Gean jim gong.
No, goeiemoarn. Sis it ris.
Goeiedei. Ja, sa'n fjouwer maand lyn hie ik, ja, flink longcovid te pakken. Siet ik der even goed út. En no, flink koarts en gryp, op bêd. En mar ja, it bliuwt in bytsje, in bytsje hingjen. Ik ha dus twa wiken al op bêd lein en no ja, no is it eigentlik net sa, ik wit net sa de hâlding sis mar.

En no, ik wurd hieltyd rap wurch en sels boadskippen dwaan is my, my te fier. Ja, op it wurk al gau wurch en dan, ja, moat ik mar wer op 'e bank, dan bliuwt it echt in bytsje hingjen. En as ik sporte moat, ik moat der net iens oan tinke. Dan, oan 'e iene kant tink ik fan ja, ik wol wol wer fit wurde, mar no ja, it is my echt te swier. En no ja fan dy simpele dingen dy't ik earst hiel leuk fûn, tink ik fan no even net, want ik kin it der noch net by.
It is dy allegear te folle.
Ja. It, ik wol eigentlik wol even witte wat der oan 'e hân is.
Dat snap ik. En uh, do seist twa wiken flink siik west, dus dan bist ek aardich, hiest it aardich te pakken. Uh, en uh, yntusken bist wol wer út bêd, dus der is wol in foarútgong west.

Ja, want watfoar wurk dochst?
Ik wurkje gewoan yn 'e supermerk.

En bist alwer in bytsje oan it wurk of noch hielendal neat?

Nee. Dat wol noch net?
Ik ha wat lêst fan it ademjen
Ja. En hast natuerlik ek astma, dus dat helpt net, net mei yn it herstel.

En welke pufkes brûkst op dit momint?
Uh, salbutamol hjit dat blauwe dinkje.
Ja, dat blauwe dinkje. Oké, en dat is de iennichste dy'tst op dit momint brûkst? Ja. Hé, en ast gewoan hjir mei my praatst, ha ik net de yndruk datst benaud bist?
Nee, dus dat skeelt ek wol wer.

Oké, en it treprinne, hoe giet dat?
No, dan moat ik wol even, ja, it giet wol, mar
Moatst bovenoan wol bykomme.
Ja, dan moat ik wol even sitte. No ja. Krekt as yn sa'n flatgebou ofsa, no, myn beppe wennet dan yn sa'n flatsje. As ik dan hielendal omheech rinne moat, no, dan moat ik wol even pauze hâlde healweis.
Ja, se ha noch gjin lift dêr?

Nee, nee. Oh, dat falt net ta dan. Ja, sjoch, dat heart natuerlik net. In jongkeardel as dy, dy heart gewoan dy trep op te draven. Uh, mar dat, dat slagget net begryp ik. Uh, hoe is it mei it iten en drinken?
wol wat, dat is wol te dwaan hear.

Ja. En yn sa'n mate datst eigentlik neat fan dy gewoane dingen dwaan kinst? Want do seist.